Sa, goeiemoarn. Jo binne hjir kaam omdat jo fragen hiene, omdat jo bang wiene foar heech golesterol. Kloppet dat?
Ja, dat kloppet.
Ah. Ik sjoch hjir wol in oantal saken. Normaal ha jo yn it ferline probearre ôf te fallen op meardere, meardere kearen. Hoe is dat in bytsje gien?
No, inderdaad meardere kearen besocht, mar uh, ja. It uh, it foel my nochal swier en uh, ja. It giet net fansels yn alle gefallen.
Nee. Min om te hearren, mar goed dat jo it wol dogge.

Dat jo jo der wol goed foar ynsette. Uh, ja, jo wolle, hiene ek de fraach dat jo graach in hertfilmke woenen en uh, in bloedûndersyk ha woenen.
Ja, ik twivelje sels in bytsje fan uh, want ik ha it ek wat yn 'e famylje sitten en uh, ik tink fan no, ik moat mar ris even nei de húsarts om te betinken oft der miskien wat, no ja, te sjen is op in filmke of uh.
Nee, inderdaad. Want sjoch, we kinne sawiesa wol eventsjes in bloedûndersyk dwaan want oansjoen jo gewicht, jo binne wol ja, wat steviger, om it even oars te bringen, hûndertfiventritich kilo. En dan is it faaks wol even tûk as we toch even in bloedûndersyk dogge.
Liket my wol goed.
En uh, dêrneist ek in hertfilmke. Ja, dat is uh, ek yts wat wy wol dwaan kinne. Foarnaamlik ek fanwegen jo heit, dy't op achtenfjirtichjierrige leeftiid in hertoanfal hân hat.

Dat sit hjir ek yn Ljouwert en it sit neffens my yn dy grutte glêzen piramide, sit it neffens my noch altyd.
Kloppet. En dan kinne we dêr ek nei it sikehûs, dus uh.
En dalik ek noch, ek noch yn it sikehûs ja. En uh jo hiene ek noch wat fragen oer golesterol sels.
No ja, binne der ek oare manieren, ja, as it konstatearre is dat it it is, hoe't ik dat sels op ien of oare manier mei iten of drinken ferbetterje kin? Of ferleegje kin?
No ja, foarnaamlik goed wetter drinke, dat is sawiesa ientsje dy't fan belang is. En ek oppasse mei it iten, dus ja, in bytsje sûner ite. Dus uh, minder maklike maaltiden, minder uh, ek minder saken fan de snackbar ha of fanút de frituer. Want dêr sit bêst wat fet yn, want it golesterol, dat is nammentlik, dat is fet. En uh ja, hast ek in goede soart golesterol, dêr kinne jo, dêr meie jo wol mear fan ite. Dy sit faak wat mear yn fisk, dat hjit uh, hege tichtheid golesterol, dy is sûn foar jo, en dan hast ek noch de lege tichtheid golesterol en dat is foar, dat is faak de golesterol dy't mear yn it ûnsûne iten sitte. Dus as jo it ûnsûne wat mear mijde en dêryn it plak foar, ja, wat mear grientes en de ja, de normale, de gewoane ierdappels, griente en fleis pakke, dan sitte jo dêr sawiesa goed mei.
Oké. Ha jo dêr ek ja, in bryfke foar? Jo fertelle it my no, mar miskien uh, wit ik it letter net mear.
Ik ha sawiesa yn, yn 'e wachtkeamer, sil ik wol even freegje oft jo in pear bledsjes meikrije sadat jo goed lêze kinne en dan kinne je it op in rêstich plak even goed útfine kinst.

Ja, kloppet. Ja.
Sa. En jo hiene ek noch in pear fragen oer erflikheid kwa golesterol, hie ik meikrigen. Want jo hienen ek susters dy't beide ek lêst ha fan in heech golesterol?

Der uh, der sit inderdaad wol in link mei heech golesterol en dan wol de slechte golesterol. Mei hertproblemen. Want dêrfan kinne jo fetten tichtslibbe. Om it mar even wat maklik út te lizzen, dyn ieren binne, dat is de túnslang. Allinnich dyn túnslang dêr komt in lyts ophopinkje sitten fan uh, plakkerichheid en dat is dus te folle stront, dat komt derop te sitten en dat soarget derfoar dat it bloed minder troch de ieren rinne kin en dat kin, foarnaamlik by it hert, kin dat derfoar soargje dat jo in ynfarkt krije kinne, want dan kinne jo it net mear.
Nee. Of yn 'e longen of yn
inderdaad ek, mar it meast foarkommende is faak wol it hert.
Ja. Oké.
En der is wol in uh, erflik komponint oan heech golesterol.

En dat hoecht net per se te wêzen omdat jo sus it hat, dat it gelyk erflik is. Mar it is hiel folle linkt oan de, oan faak in ûnsûne levensstyl.

Ja. No ja, dan kinne we ek, kinne we even sjen nei allinnich myn lichem. Ik bedoel as ik it al ha, dan makket it net safolle út as myn susters it ek ha natuerlik. Nee.
No ja, we kinne dus even sjen. Jo hiene ek in fraach oer hoe't jo it omleech krije kinne. Sûn ite, dat klinkt wol tagelyk hiel breed, mar dat uh, ja, is gewoan eigentlik in bytsje in kwestje fan eventsjes wat minder faak nei de snackbar ta, it bierke even stean litte.

En ek bewege. Dat helpt ek. En ja, ik gean net fan jo freegjen bygelyks Begjin stadichoan dus. Uh, begjin mei eventsjes in pear kear in blokje om te gean en dan steeds fierder te gean, steeds fierder op te bouwen. En fanút dêr trochgean. Moatst altyd ergens begjinne. Even sjen, ha jo noch mear fragen oan my?

Nee, it rikjen, it rikjen hat minder effekt op it golesterol, mar it is net goed foar de, foar de ieren, want dêrtroch kinne se ek ticht, beskadigd rakke en tichtslibbe. Dus it is ek, ek handich om dêr ek nei te sjen. Want wat ik wol oanried, ik sil net sizze, ik soe natuerlik wol wolle sizze stopje mei rikje, dat is it bêste watst dwaan kinst, mar omdat jo ek uh, natuerlik aardich oergewicht ha en jo wolle earst even de kondysje opbouwe en net twa dingen tagelyk dwaan. Earst begjinne mei it ien en dan dêrnei mei it oare, want ast twa dingen tagelyk dwaan giest en rikje, dat is, dat is hiel ferslaavjend. Dêr komt, dat is net eventsjes yts fan en jo binne derfan ôf, dat kostet tiid en ik soe earst gewoan sjen fan earst even goed op kondysje komme, dan wurdt it stopjen mei rikjen ek makliker dêrnei.
Ja. Ja, it is in bytsje ien ding tagelyk.
Earst it ien en dan it oar. Uh, ha jo hjirneist noch oare fragen?
Ja, ja, ik ha hjir noch in ferdikking om myn pols. Ik wit net oft it hjirmei te krijen hat of dat it al is, mar ja, ik sit hjir no toch by de húsarts, dus uh.

No ja, ik doch noch wolris wat yn 'e tún Ik klus noch wolris wat. Ik bin normaal ek.
Ja, we kinne natuerlik sjen, want oergewicht dan hast faak, dan kinst noch wolris lêst krije fan jicht. Mar dat sit mear en dat sit faak mear yn 'e ankels. Ik tink dat dat it, de rjochterpols, dat dat gewoan even in kwestje is, even lekker rêst litte nimme, goed stabyl hâlde, goed rjocht hâlde, en dat it faaks oer in pear wike alwer better wêze mei. Mar it hat net effekt op, op, it hat net te krijen mei it hege golesterol.
Nee, nee. Oké. No, ik sil it wol even de kommende tiid yn 'e gaten hâlde. As it net fuortgiet, dan kom ik wol wer werom.
Uh, dan soe ik inderdaad sizze, kom sawiesa even wer werom. En as jo dêr ek lêst fan ha, dan kin ik sawiesa wol sizze, nim ek in pear parasetamol. Jo meie uh, trije kear op de dei tûzen milligram ha, dus dat binne twa tabletsjes fan fiifhûndert.

As dat net echt oanslacht, dan kinst dêrneist ek noch ibuprofen nimme. Dêrfan meist earst in piltsje fan fjouwer, in begjindosis fan seishûndert fan ha en dêrnei meist noch twa kear fjouwerhûndert ha. En dat is it. En it is foarnaamlik foar de pols even kalm oan, even lekker rêste litte. Ha jo noch oare fragen?
Uh, no ja, moat ik my op dit stuit al wat soargen meitsje, of helpt dat net? Of wurket dat tsjin?

Mar sjoen nei it gewicht en it rikjen, ik soe sawiesa sizze, probearje wol uh, nei in sûnere libbensstyl ta te gean. Want dat makket net út, dat helpt altyd.

No ja, jo, wy meitsje in ôfspraak foar jo om uh, om rinne te litten, dan wurdt it nei it lab tastjoerd en dêrnei is it faaks yn deselde wike noch wol dat jo antwurd krije.

Dan is it twa, trije dagen is it.

En dan kinne jo ek sawiesa weromkomme en dan kinne we ek de boel even trochnimme. Kinne we even goed útlizze fan wat is dit, wat is dat.

Mar jo ha, ha jo ek noch wolris lêst fan as jo de treppen opgean, dat jo dan hielendal bûten adem binne? Of giet dat noch wol, in treppen op en del?
No, de treppen op en del, dat slagget noch wol. Mar tsien kilometer rinne, dat uh, dat, dêr wurdt it liif net hiel bliid fan en de knibbels ek net.
No ja tsien kilometer, dat is noch wol in aardich ein.

Toen wie it normaal. Nee, mar as jo noch gewoan goed yn beweging binne en net echt folle lêst ha fan pine op it boarst, dan soe ik net sizze, dat jo jo hiel, hiel bot soargen meitsje moatte.
Nee, nee.
En uh, ja, probearje nei de tsien kilometer ta te kommen. Dat, dat tiids.
Lytse stapkes, dan komme we der ek wol. En uh, sa'n hertfilmke, hoe sjocht dat der ûngefear út? Ik ha wolris heard fan, fan holtes en uh.
Mei in hertfilmke, dan, it is in filmke mar we ha natuerlik gjin byld. We sette elektroanen op jo boarst, dy komme hjirre, hjirre en hjir te sitten. En dy gean uh, de elektryske ympulzen dy't nei it hert ta gean, gean dy folgjen. En dan krijst in uh, uh, even sjen, ik sil even in pinne derby pakke. Jo ha fêst wol in kear op TV sjoen dat, uh, dingen dy giet dan, sa in bytsje.

En dêr sitte wy nei te sjen en dan gean wy sjen, is dit stik goed? Is dat normaal? Sitte de ôfstannen, dit is no ientsje, normaal hast der hjir ien, moatst der dêrnei noch ien en dêrnei noch ien. Sitte dy goed fan elkoar ôf? Sit der net in hiele grutte pauze tusken? Slacht dy gjin slach oer bygelyks? En dêr sille we nei sjen en as hjiryn, hjiryn ôfwikingen sitte, kinne we sjen oft der in probleem is yn it hert.
Ja. En dat is de kardiolooch dy't dat útlêst en uh, dy jout de resultaten oan dy wer werom en uh, dy komt mei in advys? Of uh?
Ja, dy sil inderdaad de boel trochstjoere nei my en dêr sil ek in advys by sitte. As it gewoan normaal is, dan dogge we der neat mei. Sit der bijvoorbeeld in lytse ôfwiking yn, dan sille we sjen fan, wat is it eksakt en dan gean we fanút dêr, gean we fierder, fan wat sille we hjirmei dwaan.

Nee, tink dat dit wol dúdlik is. En no ja, ik sil besykje om ek wat oan myn gewicht te dwaan, dêr hoech ik net mei te wachtsjen, dus dêr kin ik no wol, hjoed-de-dei wol mei oan 'e slach.
Wat sûner ite, as jo noch allegear honger ha, wat mear griente ite yn stee fan mear ierdappels of mear fleis. Dat is sawiesa better.

En alles yn lytse stapkes dwaan, net yn ien kear tinke, we gean in heale maraton dwaan.
Nee.